Ja, goeiemoarn. No, ik ha dus, ik wie dus juster oan it tennisjen en doe krige ik ynienen, ja, hiel folle lêst fan myn linkerkût. Uh, ja, ik fielde ynienen in soarte fan tik en ik hearde ek wat knappen en dêrnei krige ik echt, ja, in hiel protte pine deroan. En ik kin ek net mear goed derop rinne merk ik no.

Ja, it wie wol echt, ik fûn it echt wol heftich, ik skrok der echt wol fan, ja.
Ja. En wie it in wedstriid of wiest oan it trainen?
Nee, ik wie oan it trainen en ik hie dus, ja, ik doch dat dus echt, ja, gewoanlik trije kear yn 'e wike, dus ja, ik fyn it no wol echt hiel frjemd dat ik dit no ha.

Nee, nee, ik bin dêrnei ek fuort stoppe. Ik moast ek even sitten gean ensa, want ja, it wie echt wol heftich.

En hast fannacht wol in bytsje sliept?
Ja, dat wol. Ik hie in parasetamol nommen foar it sliepen en dat hat tink ik wol in bytsje holpen, mar net, ja, ek net echt in protte, mar wol genôch om wol sliepe te kinnen.
Oké, ja. En hoe wie it fan 'e moarn doe'tst út bêd kaamst?
Ja, doe wie it noch wol hieltyd, murk ik wol. Ja, en ek noch net echt minder wurden en ik ha doe wol in parasetamol nommen en ja, dat hat net mear echt goed holpen, miskien omdat ik no, ja, ek oan it beweegjen bin.

Ja, ja.
Dus do kinst wol in bytsje, bytsje rinne. Uh, mar uh, dat, it giet mei name sis mar op 'e, in bytsje op 'e hak sis mar, hè?

Goed. Uh, en uh, it is it linkerkût folgens my, hè?

As ik him sa besjoch, ik, ik woe it eigentlik even ûndersykje. Uh, om te sjen wat der presys oan 'e hân is. Ik ha wol in idee, mar dat wol ik graach mei in ûndersyk even befêstigje. Uh, en dêrfoar moatst eigentlik even de sokken, de skuon en de broek útdwaan. En dan sille we ris even, even sjen.
Ja, dat is prima.

Uh, dus probearje rêstich uh, op 'e knibbels op 'e bank te sitten en dan uh, as it sear docht, moatst gewoan au sizze, mar it moat even, sorry.
Ja, nee, mar dat begryp ik, ja.

No, dat giet prima. Dus no komt links, rêstich trochademje.

No, dat die wol sear tink ik, hè?
Ja, dat die wol sear, ja.
No, wat ik tink test, is sis mar oft de foet beweecht as ik yn dyn kût knyp en beide kanten beweecht moai, dus dat betekent dat uh, de spier yn it kût sis mar, dat dy net folledich ôfskuord is.
Oh, dat is moai om te witten.
Want der sit noch beweging yn, dus dat betsjut dat der, ik tink datst in swypslach hast.

Mar net hielendal. Dus uh.
Ja, want dêr wie ik dus ek wol wat bang foar, ja. Dat it echt hielendal ôfskuord wie.

Mar dit is in hiel goede test om te sjen, is er hielendal troch of net.
Ja, dat begryp ik.
Uh, it goede nijs is, dit komt hielendal klear.
Oké. Oh, nee, dat is echt moai, ja. Ja, want ik tocht al fan ja, dit, ja, wat is dit en hoe lang bin ik hjirmei dwaande sis mar?

Hjir bist wol in pear wiken mei zoet.

Dus uh, no is it sa sis mar, dat ús kûtspier, dy brûke we foaral op it momint uh, dat we uh, ús teannen omheech dogge.

Uh, dus dan rekke we dy kûtspier op en dat is ferfelend, dus dy kûtspier, dy moat wat rêst krije.
Ja, en hoe kin ik dat dan it bêste dwaan?

Ja. Dat is eigentlik it bêste, want as dy, uh, hakke in bytsje omheech is, dan wurdt dy kûtspier wat koarter, en dan kriget dy wat rêst. Ast no seist fan ja, mar goed, ik fyn it ferfelend om de hiele tiid op hakken te rinnen, it oare watst dwaan kinst is uh, gelsoaltsjes keapje foar ûnder de hakken.

Uh, dy binne ûngefear twa sintimeter heech namelijk. Uh, it foardiel fan dy gelsoaltsjes is ek, dy binne hiel sacht, dus dy jouwe wat ekstra demping en dat fynt sa'n kûtspier ek ferfelend. Witst, dy gelsoaltsjes, dy moatte fansels wol ûnder beide fuotten, want oars stiest bryk. En as je bryk stean, dan sitst hjir oare wike mei ik ha it yn 'e rêch.

Ja, want ik tennisje dus echt wol, ja, no, echt folle faker, trije kear yn 'e wike ha ik al sein, en ja, hoe komt it dan no dat ik dit dan no ynienen ha?
Ja, pech. Dit is echt domme pech.

Ja. Ja, en oh ja, dat is wol wier, dus dat, want dat, ik, ja. Ik doch meastal, doch ik wol wat in warming-up, mar no wie er wol wat koarter juster dus miskien dat it dêr dan troch kaam is.
Ja, witst, achternei, it is altyd lêstich. Uh, in goede warming-up is wol belangryk om de spieren goed waarm te meitsjen en goed te rekken, dan is de kâns om dit soart dingen te krijen folle lytser, mar ik ha ek wolris minsken hjir hân dy't echt in goede warming-up dien hienen en dy krigen it ek.
Oké, dus it is wol echt pech.
Dit is echt pech. Sis mar, uh, en uh, dit is sa sis mar, uh, want ik kin my foarstelle datst dan tinkst fan goh, soe ik it oan 'e oare kant ek krije kinne? Ja, dat kin. It hoecht net.
Oké, en ha ik dêr no ek in gruttere kâns op om dat dan te krijen, of?
Absolút net.
Oké. No, dat is moai. Dus ik ha gewoan, ja, dat is dan gewoan like grut. Ja. En as ik hjir dan mei klear bin, as dit dan oer is sis mar, kin ik dan dêrnei gewoan wer, wer sporte? Of moat ik dêr dan noch even mei wachtsje?

En uh, twa wiken, uh, sis ik altyd fan no, nim sa folle mooglik rêst en sommige minsken dy ha der safolle lêst fan, dy fine it sels fijn om wat ûndersteuning mei krukken te, te dwaan. En uh, ik sil dy wol even foardwaan hoe'tst rinne moatst mei krukken dan. Uh, want dy krukken, dy moatst delsette op it momint datst dyn seare foet ek delsetst.

Sadatst de belêsting fan dy seare foet.
Dy komt dan op in kruk.

En dan meist dyn foet wol in bytsje belêste, mar dan hellest, no, ûngefear de helte fan it gewicht, setst op 'e krukken en de helte fan it gewicht op 'e foet, dus dan wurdt er wat minder belêste. Mei krukken rinne is wol yngewikkeld en muoilik, dus ast tinkst nei trije dagen, no, ik fyn it eigentlik nofliker sûnder, it hoecht net beslist.
Nee, want ik ha dus ek it idee fan no ja, it, ja, it docht wol sear, mar it is no, ik kin der noch wol op rinne. Ik merk wol dat it minder giet, mar it is wol fan no ja, ik bin ek de kommende dagen ek frij, dus ja, ik soe miskien ek sizze fan ik wol it noch wol sûnder krukken besykje.
Prima. No, ik soe sis mar net einen rinnen gean. Gewoan wat omskarrelje, yn 'e hûs dyn gewoane dingen dwaan, dat is prima. Uh, ik soe net rinnend nei de winkel gean, mar toch even de fyts pakke.

Want dan belêst.
Oh, want fytse kin dan noch wol?
Ja, fytse giet faak hiel goed.
Oh, oké.
Dus, want dan belêst dyn kût net. Wol oppasse datst op 'e rjochterfoet stapst ast ôfstapst.
Oké, oh, dat is wol in goeie tip, ja.

Mar goed, dat dochst ien kear en dan hast wol yn 'e gaten, dit doch ik net wer, hear. Want dat is gewoan net noflik. Dus dat soe ik, soe ik net dwaan. Uh, dus fytse, dat kin prima. Uh, even net sporte. Uh, dus uh, hakken oan of gelsoaltsjes ûnder de hakken. Uh, besykje wol om dy foet goed ôf te wikkeljen. En de foet goed ôfwikkelje betekent hak, middenfoet, teannen.

En uh, want ast no dernei rinnen giest, uh, en do giest der seis wiken nei rinnen, dan uh, en nei dy seis wiken moatst wer gewoan rinne, ja, dan bist sa wend oan dat ôfwikende looppatroan. Dan moat ik soms minsken nei de fysioterapeut ferwize.

Om wer normaal te rinnen.
Oh ja, mar dat is dan goed om wol goed dan om te tinken want.

Ik soe krekt sizze. Dus besykje fuortendalik goed dy foet ôf te wikkeljen, sadatst net hjir oer in pear wiken komst fan no, ik rin sa raar. Uh, en dan uh, no, sjoch even sis mar, want do bist jong en hartstikke fit, dus miskien herstelt it wat sneller ast echt normaal rinne kinst, sûnder pine.

Dan meist ek wer sporte.

Uh, as it slechter wurdt.
Ja, oké. Ja, dus it mei net no echt folle minder wurde?

Uh, dat is, faak is de earste dei giet it noch, en dan de twadde dei, dan is it faak it slimst. Dus uh, as it moarn erger is, is it net erch, mar dêrnei moat it eigentlik net fierder achterút gean. Uh, of ast tinkst fan hé, ik kin myn foet, ik kin myn teannen gewoan net goed omheech krije. Dat hoechst net hieltyd te besykjen want dat docht sear, mar ast merkst mei it rinnen fan hé, dat wol echt net, dat is in reden om oan de bel te lûken.
Oké, nee, dat is dan ek, dat is wol in moaie oanwizing, ja.

Nee, oh. Oké.

Nee, absolút net, want dat sit it herstel yn 'e wei. Dy spier moat júst de rêst krije om moai nei mekoar ta groeie te kinnen en ast it massearrest, dan kinst it júst wer losmassearje, dus niet masseren.

Moaisa. Hast fierder noch fragen op dit momint?
Uh, ja, ik sit noch in bytsje te tinken fan moat der net in foto makke wurde ofsa, want ja.
Ja, nee, in goede fraach, dat snap ik. Nee, want op in foto sjogge we eigentlik allinnich mar bonken.

En dit is in spierprobleem.

En dy spieren sjogge we net op bonken, dus uh, en witst, der is niks stikken, dyn bonken, dy binne gewoan hielendal hiel. Dus nee, in foto, dat foecht neat ta op dit momint.
Nee, oké. En in operaasje, is dat ek net nedich? Dit moat echt fansels gewoan oer?

Sjoch ik eigentlik noait.
Oké. Oké, dat is ek wol goed om te witten, ja.
Dus. Ha ik dy sa goed genôch ynformearre?
Ja, ik tink it eins wol.

Ik wit no wol genôch, ja.
Moai. Sterkte dermei.
Ja, tankewol.